Ja, goeiemoarn, it is even mei de assistinte.
Goeiemoarn, jo prate mei Jan de Boer fan Koudum. Ik belje even fanwegen myn fuotten. Dêr haw ik in soad lêst fan. Ik ha in dreech en in wurch gefoel.

En oan 'e ein fan 'e dei is dat it slimst, nei in lang skoft rinnen, nei in lang skoft stean. De klachten binne in wike as twa lyn begûn. Uh, en ik ha sels ek al even sjoen fan wat kin it wêze en ik sjoch dat de ieren yn 'e fuotten, dy binne, ja, dy wurde wat blau fan kleur. Se sjogge der wat kronkelich út en se binne wat dúdliker te sjen as dat se earder wienen.

Ja, datst dyn benen net goed stilhâlde kinst.
Nee, en dêr wurd ik echt wekker fan. En ja, jo ha fêst wolris kramp hân, docht in hiel soad sear, dus.

Frij ferfelend.

Uh, ik sjoch dat de hûd om de plakken hinne feroaret ek wol in bytsje. Dus ja, de hûd is wat read, in bytsje skulferich. Der ûntstean wat lytse wûntsjes. Uh, ja, ik wit myn omke en myn heit, dy hawwe beide ek lêst fan spatieren. Dus ik bin in bytsje bang dat ik dêr ek lêst fan ha.

En dêrom belje ik mar even.
Ja, it sjocht der sa ek in bytsje út? Wat heit ek hie?
Ja, wol in lyts bytsje. Mar ús heit hat net, hat net dy feroaringen op 'e hûd, net dy readheid en dy skulfers en dy lytse wûntsjes. Dat hat hy net, dus ik wit net oft dat slim is, dat ik dat ha.
No, dat is wol ferfelend.

No, dyn bloed streamt wierskynlik net helemaal mear goed, hè, mei spatieren. Hè, dan sitte klepkes yn 'e ieders en as dy net mear goed tichtgean, omdat de ieders wat te dik wurde, hè, dan kinne de klep noait mear goed slute, dus dan komt it bloed net mear goed omheech of goed nei beneden.

Ja, dan bliuwe de ôffalstoffen wat hingjen.

Hè, der binne ferskillende mooglikheden om spatieren te behanneljen. Se kinne se strippe en se kinne se spuitsje of uh. Brâne, ha ik ek wolris heard, dat se dat dwaan kinne. Mar goed, dat is yts wat it sikehûs wol fierder mei dy oerleit. Mar it is wol ferstannich om dêr even nei sjen te litten.

En dêr bin ik ek wol in lyts bytsje bang foar, dat ik dat ha kin.
Ja, dat snap ik. Ja.
Tinke jo, uh, oan 'e hân fan 'e klachten dy't ik no.
No, as ik dit ferhaal sa hear net. Bist net benaud, hè?
Nee, ja wol, mar ik ha ek astma, dus ik tink dat it dêr, no, dat hat dêr mear mei te meitsjen tink ik.
Ja, oké. Want dat is net mear wurden dan oars?
Nee, it is net mear as oars, nee.
Nee, nee. En dêr brûkst medisinen foar en dêr kinst it op sich wol mei stjoere?

Ja, dat is wol wat dikker as dat it wie.
En stiet dat, dat fel, want by in tromboazebeen sjochst it, hè, de hûd altyd as in hiel strak spannen glimmend been. Herkenne wy dat.

Nee, nee. No, ik tink fuort net oan in tromboazebeen, mar uh, datst even langskomme moatst, liket my wol hiel ferstannich mei dizze klachten. En hast it oan beide benen seidest, hè?
Ja, oan beide kanten.

Ik fyn it wol ferfelend.
Ja, no, helemaal want sa âld bist ek noch net. En dan is dat net, it sjocht der ek net leuk út en it fielt ek net lekker, dus.

Dat liket my hiel ferstannich dat we in ôfspraak meitsje.
Oké. En uh, spatieren, ik woe ek wol graach witte, is dat, kin soks wer oergean of bliuwt dat yn prinsipe groanysk?
Giet út sichsels net wer oer. Nee. Nee, meastal nimt it faak allinnich mar ta sis mar.
Oké, it wurdt allinnich mar slimmer dus.
Ja, dat is, teminsten, ik hear oan dy datst bêst al, hè, echt kronkeljende faten sjochst.

Dus dan binne se al aardich dik, as ik dat sa hear. Hè, de measten, dy begjinne faak hiel lyts, mar toen hasto der noch gjin lêst fan hân en it is dy net opfallen, mar no'tst der echt pine oan krijst en sjochst dat de ieren sa opsette, mar no'tst der echt pine oan krijst en sjochst dat de ieren sa opsette, ja, dan bist alwer in stapke fierder, dus.
Ja. En se jokje dus ek hiel bot.
Ja, no dat wol allegear wol. Dat heart der allegear wol by.

Ja, dat snap ik. Mar ja, ast der hiel bot oan jokkest, dan hast drekst de boel iepen.
Ja. Ja, dan ha we in probleem.

Dus jo moatte mar net te lang wachtsje, want eventueel kin dokter dêr miskien noch wol even wat salve foar jaan.

Hè, dus.

Ja. Dat liket my dan wol ferstannich.

Oké. En dy sjocht dan fierder.
En dy ja, dy docht allegear wer testen en fanút dêr wurdt dan besluten watfoar plan der fierder makke wurdt. En dat kin in operaasje wêze, mar dat kin spuitsje, dat is mar krekt wat hy it ferstannich fynt om te dwaan.
Ja. Ja, myn heit en myn omke dy hawwe it dus ek.

Binne spatieren erflik? Kin ik, kin it wol dat it yn 'e famylje sit, of hat it der miskien mei te krijen, sjoch, ik beweech eins as ik earlik bin ek net genôch en ik ha in kantoarbaan dus ik sit in soad.
Sitst ek in protte, ja.
En ik gean wol gauris tusken de middei even in blokje om.

Nee, fierder bist ek net ien dy't sport?
Uh, ja, no ja, bytsje wat loaiige sport, tafeltennis sis mar.

It moat my net te folle beweging kostje.
Nee, mar bewege is wol goed, hè. Want hoe better dat bloed streamt, ja, hoe better dat natuerlik is foar ús. Dus dat soest miskien ek noch wer wat oppakke kinne, om wat mear te bewegen. Dat is sowieso goed. En it gewicht, hoe sitst mei dyn gewicht?
Ja, yn prinsipe ha ik wol in sûn, sûn gewicht.
Moai, goedzo.

Ja, ús heit draacht sawiesa hoazzen.
Ja, ja. Want dat soe miskien ek noch wol wat wêze, hè, datst seist fan dan lûk ik dy fêst oan.
Fyn dat toch altyd wol wat foar in âld man.
Ja, dat begryp ik.
No, en ik bin sels noch mar twaëntritich.

Dan tink ik ja, moat ik dan, want it wurdt drekst ek simmer en dan yn 'e koarte broek oer strjitte mei hoazzen.
Nee, dat liket, nee, dat begryp ik ek wol. Mar asto seist, hè, ik sit op kantoar en dêr draachst fêst net in koarte broek.

Hè, en dan soest yn dyn wurktiden dat wol dwaan kinne.

En wat dogge dy steunhoazzen eksakt?
No, dy jouwe ek druk oan 'e bûtenkant. Hè, want der is natuerlik in protte druk oan de binnenkant en asto dan dat wat steunst fanôf bûten, dan ha de faten it wat makliker en krijst ek wat minder klachten derfan.
Om makliker te sirkulearjen sis mar.
Ja, ja.
Oh ja. No, as ik dat sa hear fan druk fan binnen en druk fan bûten, dan bin ik hast bang dat de boel ymplodearret, mar dat sil wol in bytsje tafalle.
Ja, dat falt seker ta. Ja hear, dêr hoechst dy net soargen oer te meitsjen.

En dy binne net sa djoer?
No, dat hinget derfan ôf welke soart ast nimst. Hè, do hast ek wer alderlei ferskillende priisklassen, hè, mar ast echt aangemeten kousen krijst, dat hoecht foar no noch net.

Nee. Dat hoecht net, do kinst no earst sels wol even in pear helje.
Ja. Jo tinke wol dat it goed is om even del te kommen by dokter?
Ja, want do joust echt dúdlik oan, hè, datst der behoarlik lêst fan hast en do kinst se goed sjen, dus dat is wol yts uh, wêr't even nei sjoen wurde moat en in trochferwizing.

Oké. En ik sliep ek sa min omdat ik dus in soad, ja, wekker lis fan 'e krampen nachts. Mei ik ek slieppillen nimme dêrfoar? Of sizze jo dat is net tûk?
Nee, dat is dêr net foar bedoeld, nee.

Oké. Better fan net dus.

Hè, dan falst miskien goed yn sliep.

Dat mei gerêst. Hè, mar foar no uh, do kinst oer in pear dagen wol komme, dus dan hast yn ieder gefal ek even by de dokter west en dan kin de húsarts ek even mei dy oerlizze watfoar mooglikheden der binne. En hè, freegje him dan ek noch even fan goh, as ik sa lang wachtsje moat foardat ik nei de spesjalist kin, is der dan noch in piltsje dat ik miskien nimme mei?

Hè, dus, moatst der echt even foar langskomme.
Oké, dan doch ik dat.
Goedzo.
Uh, wannear, wannear kin dat it bêste?
No, nije wike, lukt dy dat?
Ja, ik kin nije wike wol.
Ja? Nije wike tiisdei?
Ja, tiisdei is prima.
Ja? No, dan dogge we it nije wike tiisdei om kertier foar tolven, is noch in gatsje.
Dat is goed, dan bin ik der dan.
No, sjogge we dy dan.

Ja hear, doeg. Sa ha we toch wer hiele oare petearen, hè?